No, blurren, dêr wiest alwer.
Ja, dêr wie ik alwer.
Ja. Wat skeelt deroan?
No ja, ik ha al twa jier lang hieltyd mear lêst fan it sykheljen en dat is natuerlik wol hiel ferfelend, want ik fiel my hiel benaud. It jout in hiel benaud gefoel. En ja, as ja, as ik sykhelje, dan hear ik it soms in bytsje piipjen, dus dêr makke ik my wol hiel erch soargen oer eins.
Ja, no, dat kin ik my foarstelle. Hè, seker omdatst it earder net hiest. En uh, binne der ek dingen feroare, yn dyn omjouwing of yn dyn deistich libben? Datst seist fan no, hè, uh, toen is dat begûn.
No, ja, in moanne lyn moast ik bêst wol in soad hoastje ek, mei slym. Dus toen echt wol in bytsje ferkâlden eins. Uh, en it hoastjen waard ek hieltyd slimmer wannear't ik my mear ynspande. Uh, sa as it sporten. Ik bin bêst wol sportyf. Uh, en ja, it soarget derfoar dat ik gewoan hiel faak wurch fiel en dat ik ek minder sporte kin, wat natuerlik hiel ferfelend is.
Seker. En hè, ik frege niiskrekt fan oft der ek wat feroare wie, want is it yn 'e simmer begûn of yn 'e winter? Makket dat noch út, it seizoen sis mar?

Uh, mar ja, twa jier lyn begûn it en ik krige der hieltyd mear lêst fan eins.
Ja. En uh, dy heakoarts, dat is meastal yn 'e simmerperioade, bist dan ek wolris benaud? Of is dat mear wat prúste en in bytsje rinnende, triennende eagen en in loopneus sis mar?

Mar gjin, net benaud op 'e longen?
Uh, ik ha wol hieltyd, it is, sa't ik al sei, twa jier lang, it sykheljen is lêstich, mar ik wit net oft dat troch de heakoarts komt, mar ik ha it wol.
No, wierskynlik net, hè, want dat is bûten it heakoartsseizoen, dus dêr sil bêst noch wat oars ek oan 'e hân wêze. En hast yn dy tiid bygelyks ek uh, húsdieren krigen? Hûnen of katten?

Hè, of bist ferhuze? In oare omjouwing? Bist op keamers gien, of?
Ja, ik bin wol yn in oare omjouwing kaam, dus dat soe wol kinne, mar ik wie der wol, ik wit net oft, ik tink dat it miskien astma wêze kin, want beide myn âlders ha ek astma.

En ja, ik wit eins net wat it oars wol wêze kinne soe.
Nee.
En ja, ik brûk der gjin medisinen foar ofsa. Wol, ja, noasspray ha ik foar de heakoarts mar ja, it kaam en ik ha der lêst fan, dus ja, toen gie ik mar nei de húsarts.
Dat is inderdaad terecht, hè, want dan kinne we sjen, hè, terjochte, even sjen oft we dêr ek wat oan dwaan kinne. Hè, sadatst dêr wat minder lêst fan hast.
Ja.

Ja, wy ha wol in famyljeskiednis mei astma, ja.

Uh, nee. Ik rook net, nee.
No, ek noait oan begjinne. Seker mei dyn gefoelige luchtwegen, sowieso in min idee.

Binne der noch oare dingen dy't ik vermijden moat?
Uh, ja, ik wit net, hoe sjocht dyn hûs derút? Hast bygelyks uh, stoffen uh, in stoffen flier, tapijt op 'e flier of stoffen gerdinen? Of is it allegear moai glêd bygelyks?
Wy ha in glêde flier, ja.

Oké. Hè, want ik wol jim net op kosten jeie. Hè, mar it is wol wichtich, hè, as jo uh, astma ha, hè, om dan, faak is it dan in oergefoelichheid foar huisstofmijt, hè, om dan safolle mooglik glêde flieren, in glêde rútbeklaaiïng te hawwen.

En ek regelmatich stofsûgje. En bygelyks, as it, bêdeguod regelmatich wikselje, en dan ek even waskje op sechtich graden. en net op tritich of fjirtich graden. Hè, dêrmei kinne je huisstofmijt ek wat, hè, uh, ferminderje sis mar. En fierders is it wichtich om uh, hè, wol bliuwe sporten. Hè, ast tidens it sporten lêst hast, hè, dat neame we ek wol ynspanningsastma, hè, ik sil dy aanst in pufke foarskriuwe en ek noch even útlizze hoe't it allegear wurket. Hè, mar dan kinst bygelyks dat pufke ek brûke foar dat sporten. In healoere of in kertier foar it sporten, ast dan even sa'n pufke nimst, dan wurdt it sporten ek makliker en dan wurdst minder benaud by it sporten.

Allinnich noasspray eins.
Allinnich noasspray. No, sjoch, wat we noch dwaan kinne, hè, op dyn leeftiid dogge we faak ek noch wat ûndersyk om te sjen, hè, wêr oftst oergefoelich foar bist. Oft dat de huisstofmijt is of bisten of dat soart dingen. Hè, en dan kinne we ek sjen oft der bepaalde dingen binne, hè, yn dyn omjouwing, hè, dy't we net mije kinne. Hè, dan soest eventueel ek noch in piltsje uh, tsjin allergy brûke kinne en dan kinst dêr ek noch wol wat wille fan ha. Hè, mar de basis moat eigentlik wêze, hè, datst ek wat pufkes brûkst. Hè, en we sjogge wol faker dat it begjint, hè, mei in gewoane ferkâldheid. Hè, sa klinkt it ek in bytsje, datst toen wat mear hoastje moast fan it slym, dat soart dingen. Hè, uh, mar dat it in reaksje is, hè, op in ferkâldheid of in luchtweginfectie en datst dan dêrom benaud wurdst. Hè, dus yn 'e takomst is it ek wol wichtich dat ast wer ferkâlden wurdst en do hast in perioade, hè, datst mear benaud bist en do kinst it net mei de pufkes ûnder kontrôle krije, hè, datst dan wer even bellest mei de assistinte. Hè, want dan moatte we even dy ûndersykje. Hè, even harkje nei de longen.

Want dan kin it wêze datst noch oare medisinen nedich hast. Hè. Hè, en ik stel ek foar dat ik aanst dy even ûndersykje, hè, om te sjen oft der op dit momint ek wat spilet.

Oké. Dankewol. Dan dogge we dat.

Ja.
Oké. No, dan meist wol even it shirt útdwaan.

Hè, en even op de ûndersykstafel sitten gean, dan pak ik myn stetoskoop der even by en dan gean we even harkjen. Hè. Uh, ik set dan de stetoskoop earst even oan de foarkant fan it boarst want ik lústerje ek altyd even nei it hert. No, dat klinkt gewoan goed blurren, en dan lústerje ik no even nei de longen, dus dan meist wol even omdraaie.
Is goed.
En dan set ik de stetoskoop even, lústerje ik earst even oan de rjochterkant fan de langen en dan de linkerkant fan de longen. En dan meist wol even in pear kear djip suchte. Ja. Sucht noch mar in kear. En noch in kear links. Links. noch in kear rjochts. oké. No, op dit stuit hear ik eigentlik gjin piipjen oer de longen en ek gjin tekenen fan in longontsteking of in brongitis. Hè, dus it is net sa dat der no in ynfeksje trochhinne spilet. Hè, dus we gean ús even richte. Hè, op gewoan op de astmaferskynsels. En ik stel ek foar datst noch in kear wer weromkomst, dêr makket ús assistinte aanst even in ôfspraak foar, foar echt in ûndersyk. Hè, in longfunksje-ûndersyk. Hè, want dan kinne we even sjen oft der inderdaad sprake is fan astma en ek oftst goed op de medisinen reagearrest.

Hè, dus ast dan wer komst, dan moatst eigentlik even twa dagen de pufkes net brûke, hè, want dan kinne we ek even teste fan hoe is de reaksje op de pufkes by dy.
Oké. Is helemaal goed, ja.